Goeiemoarn, dokter.
Goeiemoarn. Wêrmei kin ik jo helpe?
Ja, mei my, jo kinne my wol helpe mei myn fuotten. Ik haw, ja sûnt in skoftke ha ik wat lêst fan pine en wurgens yn 'e fuotten. En dy pine, dy is it slimst nei in lang skoft stean. Of at ik in hiel ein rûn ha, dan is it ek wol ferfelend. Ik ha it idee dat de fuotten eins wat in bytsje nei binnen ta rôlje. En, ja, dat myn fuotten ek wat platter stean as eartiids. De, no, do hast yn de midden fan de fuotten hast sa'n, sa'n soart holte, sa'n bolling.
Ja, de voetboog.
Ja. En dy liket hast wol wat fuort. Uh, no ja, en ik ha it idee dat ik dêrtroch ek wat mear muoite ha mei it finen fan it lykwicht. Myn rinnen wurdt dêrtroch ek wol beynfloede, myn rinpatroan sis mar.
Ja. En hoelang ha jo dêr al lêst fan?
No it is eins in bytsje ûntstien, ik ha twa jier lyn myn foet brutsen en dêrnei is it eigentlik in bytsje kaam, neidat myn foet wer út it gips kaam. De, ja, ik tink dat it doe eins in bytsje kaam is.
Dus twa jier ferlyn is it, ja. En is it ek oan beide fuotten? Of is it ien foet?
Ja it is oan beide fuotten. Mar ik ha mar ien foet brutsen.

Dus ik wit net oft it dêr ferbân mei hâldt, mar doe is it eigentlik wol in bytsje kaam. Mar ik ha doe natuerlik wol in hiel soad stilsitten, want ik hie myn foet hie ik seis wiken yn it gips. Ja, dan sitst, dan sitst stil en dan rinst net, mar dêrnei is it wat ûntstien.

Ja, it wurdt hieltyd slimmer, ik kin hieltyd, no ja wat ik sis, hieltyd minder goed myn lykwicht fine, dus ik tocht ik moat der no toch mar in kear mei nei ta. Miskien is it wat oan de lette kant, mar, better let as net.
Ja, nee, dat is absolút better let as net. Uh, dus al twa jier der lêst fan en wat hat jo hjoed besluten om no hjoed te kommen?
Uh, no, it beheint my ek wol op myn wurk. Wurk, want ik wurkje yn de hoareka. dus in soad, ik stean eigentlik hiele dagen en ik rin in soad. Uh, kilometers en kilometers op in dei, seker no't it yn de simmer is, dan sit it terras altyd fol dus dan bliuwst, bliuwst mar oan it rinnen. Nim al paracetamoltsjes, fjouwer kear deis twa fan dy, twa fan dy dingen. Uh, mar ja it hellet noch net in hiel soad út. No ja wat ik sis, ik sit no in wike thús mar ik wol wol graach oan it wurk. Uh, en ik hie tocht nei in wike stilsitte dan hawwe de fuotten wol wat rêst hân. Hân, en dan sil ik wol, dan sil it wol in ein better wêze, mar dat is noch net sa.
Nee. Nee. Dat is wol ferfelend, dat it der net better op wurden is. Sels mei de rêst net. Uh, even sjen hear.
En wêr tinke jo dokter dat ik lêst fan ha?
Dus dat je net mear op je hiel en de, en de, no ja teannen en sa rinne, mar dat, dat je echt op de hiele foet rinne. Uh, de foet is dêr net foar makke om op dy manier te rinnen. Dus dan krije je dus dat al it, alle spieren en de pezen yn 'e fuotten, dat dy oars samenlûke. en, no ja, sa is de foet net bedoeld om op te rinnen. Dus dan krije je ek sneller lêst fan dat je, dat je rinne en stean. Dus dan is it, makket it ek wol dúdlik dat je dan, at je de hiele dei stean en rinne, dat je dan sloopt binne oan it ein fan de dei want je stean noait sa't je hearre te stean. Dus dat is hiel ferfelend, om op dy manier de hiele dei wat te stean.
Ja. Ja, ik miende altyd, want ik ha hjir wolris fan heard, mar ik miende altyd dat platfuotten, dat dat eat is dêr'tst mei berne wurdst. Ik wist net dat dat op lettere leeftiid noch bestean kin.
It kin wol op lettere leeftiid noch ûntstean. We sjogge it faker inderdaad by bern, dy it, dy it ha. Uh, dan wurdt it faak oplost mei steunsoaltsjes, of mei trainingen om dy spieren en dy pezen wer goed te krijen. Uh, by âldere minsken, dus by folwoeksenen dêr wurket, no ja de oefeningen faak net sa goed mear mei, it is echt minimaal tot oant neat oan ta. Dêrfoar hawwe we faak noch wol in operaasje dat we dwaan kinne.
Okee, in operaasje.
Ja. Dus ik wit net hoe jo dêrnei sjogge.
Ja, wat soe dat úthelje, in operaasje?
Uh, dan kinne se de bonken en alles wer goed delsette, en at je dy hiele voetboog wer werom krije, en dat je dan, no ja, nei it herstel, dat jo gewoan wer goed rinne kinne.
Okee, dus jo sizze at ik sa'n operaasje doch, at ik dêrfoar kies, dan soe ik dêrnei wol wer itselde rinne kinne as dat ik eartiids die.
Uh, ja at de operaasje goed slagget dan wol.
Okee, en is dat in risikofolle operaasje?
Uh, dat wit ik net sa goed. Neffens my net hiel risikofol. uh. Ik bin der net yn spesjalisearre dus ik soe jo dan ek trochferwize nei in spesjalist dêrfoar. dy't, de ortopedysk sjirurch dy't, dy't, dy't dat oplosse. Dy hat der ek mear erfaring mei, dy hat it, hat it ek earder dien en dy wit ek wat de komplikaasjes dêrfoar binne. Binne en dy kin jo dêr dan wol mei fierder helpe. dus at jo tinke fan no, dat liket my wol wat dan kin ik de trochferwiziging meitsje.
Ja. Ja ik moat dêr fansels al even oer neitinke, ik wit no net fuortendaliks oft ik dat wol. Uh, mar ja oan de oare kant tink ik ja sa kin it eigentlik ek net fierder, sa't it no giet.
Nee want jo slikke ek al acht paracetamoltsjes op in dei, dat it al bêst in soad, dêr soenen jo wol in soad klachtefermindering foaral pine fan moatte ha, dat it in stik minder sear docht.

Ja it binne, it binne wol, ja it binne wol serieuze klachten. Tinke jo dat it ek ferbân hâlde kin mei dy brutsen foet dy't ik hân haw?
Ik tink wol dat dat kin. Sis mar dat je dan sa lang yn it gips sitte, en dit foet net sa goed brûke, en de oare foet moat it opfange, dan kinne je krekt de spieren en pezen krekt wer wat oars brûke dan dat it, dan dat it heart en dan gean je toch krekt wat oars stean. Ja en dan kin it wêze dat it steeds wat slimmer wurdt en dat it steeds platter wurdt. En je probearje dan goed te rinnen, allinnich ja dan brûke je de spieren wer ferkeard en dan gean je noch wer ferkeard rinnen. Der kinne je ynherint sels neat oan dwaan op dat momint, dat moatte je dan ek mar krekt witte. Witte, mar it soe wol kinne ja.
Ja. Jo sizze, oefeningen helje net in soad mear út?
No, út de wittenskip blykt dat dat net in hiel soad by, no ja folwoeksen minsken net sa hiel folle sin mear hat. Jo kinne it wol probearje, mar de kâns op slagjen is net sa hiel heech.
Okee. Ja. En, spesjale skuon en soalen?
Ja, steunsoaltsjes dat, dat kin ek wol helpe yn 'e skuon. Mar dêr wurde de platfuotten sels net better mear fan. Mar dat kin wol foar dat je wat langer stean kinne of dat jo wat langer rinne kinne, dat it wat komfortabeler wurdt om te stean en te rinnen. Dat kinne je der wol út helje.

Ja, ja. Dus dat je steun krije op de punten wêr't je it nedich ha.
Ja. Okee. Dat is faaks noch wol in idee, want sa'n operaasje dêr sil wol in wachttiid foar wêze?
Ja der sil sowieso in wachttiid foar wêze, jo moatte earst noch op gesprek komme. No ja dus wachttiid, in gesprek, dan moat de operaasje noch ynpland wurde dus ja dan binne je ek sa wer in grutte tiid fierder.

Ja, presys, dat ja en jo moatte dêrnei ek noch herstelle fan de operaasje dus dan meie jo der earst ek noch net op rinne, dus ja dan binne je ek alwer in tiid, tiid fierder. Mar ik kin sowieso de trochferwizing wol trochstjoere, dan komme je yn ieder gefal dêr op in wachtlist te stean en dat jo kinne noch altyd it gesprek no ja yn gean. En at dan blykt fan no ja dit is toch net wat foar my dan kinne jo dan altyd noch nee sizze.
Okee dus in trochferwizing is noch net definityf.
Nee it is noch net definityf.
Okee. Dus ik kin myn altyd noch weromlûke at ik dochs net wol.

Okee. Witte jo ek, at ik sa'n operaasje dwaan soe, hoe lang ik dan út de rûlaasje lis?
Dat doar ik net te sizzen. Dat is echt in gesprek dat jo fiere moatte mei de ortopedysk sjirurch. Dy kin jo dêr fierder yn ynformearje. Oer hoe en wat.
Okee. Ja dat witte jo net. Der sil ek wol fysioterapy by komme te sjen?
Ik tink it al ja. Dat is uh. Mar ja dan, meastal at je fysioterapy ha dan kinne je faaks ek alwer wat oan it wurk.
Ja. Ja. Ja, it klinkt wol oft ha ik net in hiel soad opsjes, want uh.
Ja, ja. Ja it is in drege kar om te meitsjen.

Ja, dy sille net uh. Dy sille net sa mar wer fuortgean.

Mar ja jo kinne se natuerlik wol ferminderje mei bijvoorbeeld dy steunsoalen. En jo kinne dat ek earst probearje en at it dan úteinlik net nedich is, in operaasje en jo tinke fan no ja mei steunsoalen slagget it my wol, dan. It is foaral in keuze fan wat jo sels wolle.
Ja. Ja, omdat ik, ja. Kin, kin myn platfuotten, kinne dy der ek foar soargje dat der op termyn oare klachten ûntstean yn myn liif?
Ja dat kin, foaral sis mar, je fuotten dy hâldt de rest fan je lichem omheech. En dy ha, bijvoorbeeld dy komt dan ek noch de knibbels tsjin, de ankels, de knibbels en de heupen en dy gean dan ek krekt wat oars stean. Dus it kin wol wêze dat jo dêr dan ek letter mear lêst fan krije omdat je toch moatte kompensearje mei de rest fan je, fan je lichem om goed te stean. Dus it kin wol wêze dat, dat je dan dêr ek lêst fan krije.
Ja. Dan kin de hiele brut slite, sis mar.
Ja en dat it, dat je de, de knibbels en de heupen op sa'n manier brûke wêr't it no ja krekt as de fuotten net bedoeld is. En dat it dan op bepaalde plakken sneller slyt dan dat it oars dwaan soe. Hè dan krije je earder lêst fan je heupen en fan je knibbels. Dat is dan net allinnich fan je fuotten, mar ek fan, no ja oare dingen.
Ja, ja dat moat net. Nee. Uh, no is it ek sa dat ik in bytsje oergewicht ha, haw ik altyd al hân, mar ik lies online dat dat der ek mei te meitsjen ha kin. Tinke jo dat ek?
Uh, dat soe wol kinne. Ik doar der no net in ja of in nee antwurd op te sizzen, mar it kin wol dat op it momint dat jo wat, sjoch alles, it moat wol allegear, at jo wat oerwicht ha, it moat wol droegen wurde troch de fuotten. Dus ja, dy fuotten dy moatte dan wol dat goed opfange. Op it momint dat je wol wat swierder binne dan is it wol mear gewicht ek op de fuotten. En ja dan moat, dat moat it toch opfange, en dan gean se toch krekt wol wat oars stean. En. dat is itselde ferhaal as mei dat je, wat ik earder hie, mei dat je dan krekt even wat oars stean gean, en dat it dan toch noch platter wurdt. en ja je krije dan ek sneller lêst fan je knibbels en fan je heupen en fan je.

Uh, ik soe at ik jo wie earst sjen nei steunsoalen en dêr even op rinne en sjen hoe't dat giet. Uh, om fierdere klachten net erger te meitsjen.
Nee, okee. En dan wer fierder sjen fan kin ik wer oan it wurk.
Ja, it is foaral, jo moatte it foaral sels oanfiele fan, tink ik dat ik it kin of slagget it my net. Ik kin net foar jo fiele hoe't jo jo fiele.

At jo tinke dat it helpt tsjin de pine dan soe ik dat absolút trochsette.
It kin gjin kwea.
Uh, net tefolle, net mear dan wat jo no slikke en nimme.

Dat is, dat is wol de maks dus?
Dat is, ja wat der op de gebruiksaanwijzing fan de, fan it pakje stiet, jo moatte net mear nimme dan dat wat dêrop stiet.
Okee. Want myn frou dy hat wol sein, do kinst ek wolris ien of twa mear nimme.

Okee. Dus dan moat ik mar net nei har lústerje. Dy hat ek net in medyske achtergrûn, dus uh.
Ja nee dan kinne jo better nei my lústerje.
Dan sis ik wol dat dokter, ja dat dokter it sein hat.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

Ha jo fierder noch fragen?
Ja, moat ik sels kontakt sykje mei it sikehûs? Of giet dat allegear automatysk?

Okee. Mar, en jo witte net hoelang dat duorje kin dus.
Nee, ik soe it sa net witte. Ik sil hjoed de brief ferstjoere, en dan hoopje ik dat se mei in pear wiken kontakt mei jo opnimme.
Ja, okee. Mar stel ik haw binnen in moanne noch neat heard, dan gewoan ôfwachtsjen bliuwe.

Okee. Goed. Dus dan nim ik dan wer even kontakt mei jim op en dan rêde jim dermei.

No goed, dan dogge we it earst sa. Tank foar jo tiid dokter en dan sil ik earst mar ris even goede steunsoalen.
Ja, en betterskip.
Ja, tige tank.